Goeiemoarn.
Ik bin wykferpleechkundige en ik bin belle troch jo húsarts om ris even by jo om 'e hoeke te sjen hoe't it mei jo giet. Miskien kinne jo dêr ris wat oer fertelle.
Uh, ja, ik ha kontakt mei de húsarts hân, ik bin op it sprekoere west en ik hie oanjûn dat ik de lêste tiid ferjitachtich wurd. En, ja, dat ik my ôffreegje oft ik lêst ha fan begjinnende demintsy.

Uh, lêsten wie ik by de winkel en woe ik myn boadskippen pinne. En doe bliek ik myn pinkoade ferjitten te wêzen. En doe bin ik onverrichter zake nei hûs ta gien, want ik hie ek gjin kontant jild by my. En dat is ynmiddels meardere kearen gebeurd. En ik ha ek geregeld dat ik de tiid ferjit en dat ik net goed wit.
Hoe let it is?
Hoe let it is. En ik lis ek faak dingen op it ferkearde plak del. Lêsten ek bijvoorbeeld, hie ik middeis wat iten, ha ik de tsiis yn de faatwasker dien. Sleutels bin ik geregeld kwyt.
Wat sjogge de minsken yn jo omjouwing dêrfan? Reagearje minsken oars op je, of hoe sjocht dat derút?
No, myn man kin wol wat geïrriteerd reagearje as ik de sleutels bijvoorbeeld wer ris kwyt bin. Ja, en yn gesprekken merk ik wol dat it lestich is om soms de reade tried te bewarjen en ik tink wol dat minsken dat merke, ja.
Sprekke dy dat ek út? Okee. Merke jo ek feroaringen yn jo stimming?
Ja, dat, ja. Foarhinne wie ik aardich stabyl en de lêste maanden merk ik wol dat myn stimming wol kin wikselje. Dat ik it iene momint gewoan rêstich en kalm en tefreden bin, en it oare momint, ja emosjoneel.
Ja, ja. Liket my erch yngewikkeld.

Ja, ja. At jo no sjogge nei de dagen, hoe't dy ferrinne, de dingen dy't jo thús dogge, wat binne dan de dingen wêrfan't jo sizze dat giet eigentlik hiel erch goed, en dat binne de dingen dy't ik, no, lestiger fyn om te dwaan.
Uh, no ja, de dingen dy't goed gean binne de dingen dy't yn in bepaalde struktuer sitte, dus, wêrfan't dúdlik is, sa dogge we se altyd. En no ja, dat sit by my ek noch wol goed tusken de earen dus dan slagget it ek wol om it sa te dwaan. Dus we hawwe wol in daagliks ritme, dat lukt wol om dat oan te hâlden. Mar goed, wat ik ek krekt ek al sei, soms is der dan sa'n momint, ja, dat we dan tusken de middei in broadsje iten hawwe en dat ik dan it belis op it ferkearde plak set. Dus yn prinsipe, ja, it oanhâlde fan de struktuer dat lukt wol goed, allinne der binne fan dy dingen dy't te meitsjen hawwe mei plak, of de tiid, dy't dan net goed slagje.
En hawwe jo dat op dat momint troch?
Nee, earst net. En faak wiist myn man my derop. En op it momint dat hy it seit, dan tink ik wol fan, och, gut. En dan wit ik ek wol wêr't it heart te stean, allinnich op dat momint, ja, dan bin ik der blijkbaar mei de holle net by.

No, ik fyn it wol verontrustend. Want ik wit ek wol dat at it demintsy is, dan wurdt it net better. Of sterker noch, dan wurdt it allinne mar minder, oer de tiid.
Meitsje jo jo soargen oer de takomst?
Ja. Ja, ik bin no trijentachtich en ik hoopje toch noch seker wol in aantal jierren mei te gean, mar dat soe ik it liefst wolle yn goede gesondheid en mei it kopke derby.
Uh, binne der minsken yn jo famylje dy't te meitsjen hawwe mei demintsy? Mei in foarm fan demintsy?
Ja, myn beide âlders hawwe op hege leeftiid demintsy krigen.
Ja. En hienen dy, at je sjogge nei demintsy, want demintsy hat natuerlik ferskillende foarmen, de meast foarkommende is Alzheimer, is dat yts wat jo bekend foarkomt dat jo.
Ja, myn beide âlders hienen inderdaad Alzheimer demintsy.
Ja, en erflike oanleg kin meispylje, dat hoecht net altyd. Leeftiid is in belangrike faktor dy't meispilet en leefstijl kin dat seker ek beynfloedzje. Uh, at jo no sjogge nei hoe fit oft jo binne, wat sjogge je dêryn? Binne jo iemand dy't aktyf is, roke jo bijvoorbeeld ek, brûke jo medisinen ergens foar?
Uh, no ik pynstilling foar in ferslitene heup. Ja, dat is ek ferfelend. Ja. Ja dat is seker wol ferfelend. Uh, mar ûndanks dy heup ha ik in reedlik aktyf leven, sawol fysyk as mentaal. Ik lês daagliks de krante, al giet dat de lêste tiid ek wat minder, it kostet my wol muoite om de kop derby te hâlden en my te konsintrearjen. Ja, spultsjes. Puzels. Sudoku's. Kryptogrammen. Je. Je soenen sizze, dat hâldt de geast inderdaad wol skerp.
Ha jo ek medisinen dy't jo bijvoorbeeld brûke foar hege bloeddruk, of foar.
Nee, dat soart medisinen brûk ik net.
Nee. Allinnich pynstillers foar jo fersliten heup. En watfoar pynstillers brûke jo dan?

Ja, liket my in goed idee. Hé en at jo no sjogge nei wat jo oer de dei ite. Wat ite jo sa oer de dei? En wat drinke jo?
Uh, no ik begjin moarns earst rêstich oan mei in kopke kofje. En dan wat letter dan yt ik twa broadsjes. En rûn de middei dan trije broadsjes, letter yn de middei faak in gleske sûpe of molke. Middeis wat fruit en nochris in kear kofje. En jûns gewoan waarm iten.
Ja. Uh, even sjen hear. At jo sjogge nei de minsken om jo hinne. Binne der minsken om jo hinne dy't jo helpe? By bepaalde dingen? Yn de wike?
Nee, myn man en ik rêde ús samen frij goed. Behoarlik selsstannich. Us dochter komt wolris lâns foar it gruttere himmelwurk. En at der dingen ferhuze moatte wurde, of grutte dingen ferpleatst moatte wurde, dan komt ús skoansoan faak wol helpen.
Ja. En hawwe jo hjir op de buert ek goede kontakten, hawwe jo kontakt mei buren.
Ja, we wenje op in lyts streekje en we hawwe wol goed kontakt mei de buren. Dy kinne we gerêst freegje om ris mei it ien en oar te helpen.

No ja, dat der op fêste tiidstippen fêste dingen gebeure. No wat ik jo al sei, dat ik moarns begjin mei de krante, dat we rûn in oere as healwei ienen middeis even wat ite, en jûns om in oere as healwei sânen dan it waarm iten. Dus wol dat der bepaalde tiidstippen fêste dingen plakfine.
Stel dat it begjinnende demintsy is, want dêr hiene jo sels wol soargen oer. Fan, is dat it, ik wit net wat de húsarts dêroer sein hat al. Dêr binne gjin medisinen foar dy't it kinne stopje. Der binne wol medisinen foar dy't it miskien wol yts soenen kinne fertraagje. De struktuer en dagritme en fêste gewoanten binne wol hiel belangryk. No dêr binne jo al hiel goed mei beuzich, mei jo puzeljen en mei hoe't jo oer de dei jo gewoanten ynbêdzje. Samen mei jo man. En fysike. En fysike aktiviteit is ek goed. Dus miskien is it goed om de operaasje te dwaan foar in keunstheup, sadat jo goed kinne rinne. En sosjaal kontakt en steun út de omgeving is ek belangryk, ondanks dat it miskien wat lestiger kin wêze omdat jo merke dat jo ferjitachtiger wurde, dat is soms ek in yndikaasje om te sizzen fan no dan hâld ik dy kontakten wat ôf. Want ik skamje my miskien dêr wat foar. Of, dus hâld ek foaral it kontakt mei buren dy't jo leuk fine. En mei famylje. En it is goed om mei de húsarts te oerlizzen fan wat soe in stap fierder wêze om te sjen wêr't we no mei te kampen hawwe. En de stap soe wêze dat jo trochferwezen wurde nei de geheugenpoli of dat je trochgean nei de geriater yn it sikehûs. En dy kin fierder ûndersyk dwaan. Fan wat is der no presys oan de hân en wat kin jo it bêste helpe yn dit proses.
Want hoe sjocht sa'n ûndersyk derút? Moatst dan in soart test meitsje? Of hoe giet dat?
Ja, dy giet mei jo it gesprek oan. En dy nimt inderdaad in oantal testen ôf. En de húsarts dy kin jo dêr mear oer fertelle fan hoe't dat presys yn syn wurk giet en ek op welke termyn dat ûngefear soe kinne.
Toch noch eventsjes it listje derby hear, om te sjen oft dêr noch dingen op stean dy't we soenen kinne beprate. Ja, we binne der wol aardich trochhinne folgens my.
Ja, dat tink ik ek. Hawwe jo bepaalde hobby's, wat fine jo it alderbelangrykst op in dei? Of yn in wike?
Uh, no op snein in stikje te rinnen mei myn man yn it bosk. Dêr kin ik altyd wol fan genietsje. In boek lêze, al wurdt dat ek wol minder.

Ja, dat is tink ik wol in goed idee.
De húsarts dy kin jo ek, of fia ús, yn kontakt bringe mei in casemanager demintsy op it momint dat de diagnoaze is steld. Dan is it ek goed om te sjen fan, hoe kinne we ús leven sa ynrjochtsje dat it it bêste past by de dingen dy't we graach wolle bliuwe dwaan. Sa as bijvoorbeeld de sneintemiddeis in wandeling yn it bosk. En de casemanager demintsy is iemand dy't spesjalisearre is en dy't mei kin tinke oer de faze fan jo leven dêr't jo yn sitte en wat je noch graach wolle dwaan. En hoe't je it ek sa lang mooglik kinne bliuwe dwaan sa't je it graach wolle dwaan.
En, uh, hawwe we dan iens yn de safolle tiid in ôfspraak mei dy casemanager demintsy? Of hoe giet dat?
Ja, dat is oan jimsels sis mar. Wat jim ek noadich binne. Ik soe advisearje om dat yn samenspraak mei jo man en mei jo dochter te dwaan. Om dat earste gesprek plak te litte finen, want sy kinne dêrby ek oanjaan wat sy wierskynlik wol noadich hawwe, om mear ynformaasje of hoe't se jo ek it bêste kinne ûndersteune, en dan is it ferfolch yn ôfstimming mei elkoar, fan hoe faak oft jim elkoar sille treffe.
En, stel dat ik no it idee ha fan hé, it giet achterút, of myn man makket sich dêr soargen oer, of ús dochter. Is de casemanager demintsy dan ek iemand by wa't we oan kinne klopje en dat dygene dat dan kin teste?
Ja, seker. Ja, en dy kin ek jo nei de juste persoan ta ferwize wat je op dat momint noadich hawwe. Dus miskien is dat wol nei de geriater wer, of is dat nei de húsarts. Mar afhankelijk fan wêr't jo mei de kampen krije.
En stel dat it no inderdaad spilet, demintsy? Ja, dan sil it op in gegeven momint noadich wêze dat ik nei in ferpleechhûs ta gean. Of yn ieder gefal nei wat mear, ja dat der mear soarch komt. En dêr binne wol wachtlisten foar, nim ik oan. Uh, spilet de casemanager demintsy dêr ek in rol yn? Kin dy dêryn yts betekenje?
De casemanager dy sjocht ek mei jo fan, stel no dat je safier yn de demintsy gean, dan soe dy ek kinne sjen fan hoe kinne we ek it ritme thús wol behâlde, mar dat je miskien nei in dagbesteding ta gean. of nei oare aktiviteiten. Dy begeleidt jo dêrhinne. En stel dat it op in gegeven momint thús net mear giet, dan sjocht dy samen mei jim ek nei wat is in passende wenomgeving. En der binne inderdaad wachtlisten foar, mar sy sjocht mei jim samen fan wat is it bêst mooglik plak en dêr komme je dan op de list te stean. En it is wol goed om dêr tidich oer nei te tinken want op it momint dat it in spoedopname wurdt dan krije je it plak dat op dat momint beskikber is. En dat is net altyd nei wens.

Dan soenen we dêr dus alfêst nei moatte sjen, as we toch witte dat dat op in gegeven momint oan de orde komt.

Ja. Jo klinke my as in ynnovative, initiatiefnemende âldere frou. Fan trijentachtich. As se allegear sa wienen. No kinne we noch yts betinke dat dêr in rol yn spilet?
Ja, want wat binne de earstfolgjende dingen wêrfan't jo tinke fan dat wurdt echt wol minder? As je demintsy hawwe. Ik bin no wat ferjitachtich en soms wat warrig, en dingen kwyt. Mar yn in folgjend stadium, hoe soe dat derút komme te sjen?
No, want we hienen it oer de struktuer. En jo hawwe der al wat yn opboud, oan de oare kant reitsje je noch wolris dingen kwyt en de tsiis yn de vaatwasser is natuerlik ek net de gewenste situaasje. En it is wol goed ek om te sjen fan watfoar hulpmiddelen kinne dêr ek by brûkt wurde.
Ja, en miskien moatte we myn man en myn dochter ek fertelle dat se gewoan daagliks beneame welke dei it is en sa no en dan ek even beneame welke tiid it is.
Ja, liket my hiel ferstannich. En jo kinne dat wol even Googleje, op hulpmiddelenwijzer.nl. En dêr kin de casemanager ek wol in rol yn spylje.